No, goeiemiddei.
Goeiemiddei, ja.
Wat bringt jo hjir by my hjoed?
No ja, dat is net sa hiel lekker allegear, mar ik ha wol al, no, ik tink no ynmiddels fjouwer dagen al wol lêst fan diarree. En ek wol slim. Dus ja, oars wie ik net kaam, mar poeh. Ik moat echt wol, no, in kear of seis, sân, acht echt nei de wc, echt flink op in draf. Oars rêd ik it net iens. En uh, no ja, uh, sis ik ek mar fuortendaliks, uh, gewoan, it is gewoan echt brún wetter, wat derút komt. It is ferskriklik. Dus uh, sa ha ik it echt noch noait meimakke. En it duorret no echt ek al fjouwer dagen inderdaad, dus ik tink, dat is net bêst. En no, dan tinkst, it giet wol oer. no, dat giet noch net oer. No, dat giet noch net oer. En uh, no, sinds earjuster bin ik ek mislik en ik bin echt ek oan it spuien. En seker hè, as ik krekt wer wat iten ha, dan moat ik wer spuie. Dus uh, no, sinds earjuster is it begûn, ja, ris even tinke, dan is it al wol, ik tink wol in kear as fiif wol dat ik spuie moast. No, dat ha ik noch noait belibbe. Echt net, net te leauwen. Dus no ja, wol even temperatuere en ik ha gjin ferheging, gjin koarts.

Uh, ik tink, sil ik no wol in bytsje heger ha, koarts tocht ik al net, mar ek gjin ferheging, fûn ik wol frjemd. Uh, ja, no, ik fiel my no langsumoan wol hiel slop en no ja, dy mislikheid bliuwt ek mar.

Ja, ja.

Ja, ha ik wol even oer neitocht inderdaad. Ja, ik wit it net, mar ik wie uh, dêr op 'e, dêr by de markt, dêr hast sa'n nije, nij restaurant en dêr ha we mei, no, mei de pinksterdagen, dêrnei ha we iten tegearre en ik hie it lêste stikje rauwe fisk dat se noch hiene. En uh, toen tocht ik al, ik wit it net. En dat is achterôf natuerlik maklik praten ensa en ik ha it restaurant ek noch frege fan goh, hè, kin dat west ha? Mar dy seine natuerlik nee, dat, dêr kin it net oan lizze, oan de fisk. Mar uh, ja, ik ha, no ja, dat soe dan dus noch wol kinne. Mar ja, se sizze dat it net kin, mar ja.
Nee, no, as ik jo sa hear, dan wol ik sowieso graach wol even jo búk fiele.

Dus dat dogge we no earst even.
Ja.

Ja, no, inderdaad.
Hè, dat it aardich tekear giet yn dyn, yn jo búk en yn jo darmen.

Jo seine al, de ûntlêsting dy sjocht derút as brún wetter.
Ja, sa slim is it.
Hè, it is echt wol hiel slim. Ha jo der ek op letten oft der ek bloed by sit tafallich? Ha jo dat ek sjoen?
Nee, ik ha gjin bloed sjoen, nee. En ik let der wol hiel bot op want no ja, ús heit is no ja, dat is wol freeslik, mar dy is oerleden oan, dy hie darmkanker. Dus ik tink fan no ja, dêr bin ik no wol bang foar. Fan hè, no ja, mei de diarree net, mar ik tink fan no ja, no, dat witte jo fêst wol, fan dat wie echt freeslik mei ús heit. ik tink oh, dat sille we toch net ha. Mar ja, tinke jo dêroan? Fan as jo sa hearre wat ik dan ha?
Nee, dêr tink ik net oan. Hè, eigentlik is it wol sa dat by, no, as jo echt darmkanker ha, ja, faak ûntstiet dat wol wat geleidelijk. Hè, dus dat, no, dit klinkt wol echt as fan de iene op de oare dei. En foaral wat jo ek oanjouwe, dat jo gewoan jo iten net binnenhâlde kinne trochdat jo tinke oan dan wer derút spuie.

Oké. No, dat uh.

Hè, en it feit dat jo heit overleden is oan darmkanker is wol reden dat jo altyd om in coloscopie freegje meie, hè? Dus we kinne altyd in darmûndersyk los fan dit, want ik tink net dat dit, dit is net yts wêrfan ik tink fan oh ja, fuort dat ûndersyk. Hè, mar dat mei wol, as jo dat, hè, dêr hoege jo no ek net oer te beslissen, mar as dat jo gerêststelt, hè, dan kin dat altyd.
Ja, no ja, der komt op in gegeven momint, der is ek sa'n befolkingsûndersyk, hè, foar uh, dus ja, dus dat duorret dan ek net mear sa lang tink ik, foardat ik dêrfoar oproppen wurd. Dus, mar dêr sil ik even oer neitinke, ja. Tankewol.
Ja, dus dat kin altyd. Hè, as ik, as ik no dit ferhaal fan jo sa hear en dan seker mei ek wat jo iten hawwe, dan soe it my net ferbaze dat it gewoan in magedarmynfeksje is, dus eigentlik gewoan búkgryp.

In hiele, ja, toch wol in ekstreme foarm. Hè, want dit is.

Ja, dus dizze klachten dy hearre der ek echt wol by.

Ja, yn prinsipe, as der yn rauwe fisk in baktearje sit, hè, dy't gewoan uh, no ja, dat it eigentlik bedoarn west hat om it sa mar even te sizzen.
Oh, bah.
Ja, dat kin. Dat soe wol hiel goed kinne.
Ja. Oké, dus, no ja, wol fijn om dat te witten. Sa fan no, dan is it yts dat, hè, dat we witte wêr't it fan komt, mar, mar it is miskien wol raar hear. Mar ik bin ek wol bang foar wjirmen, dat ik dy ha. Ik wit net, mar ik tink toch fan hè, miskien ha ik dêr in kear programma oer sjoen ofsa, mar ik wit net, mar ik bin dêr no hieltyd bang foar.
Ja, ja.
Omdat it liif sa raar reagearret.

Nee, ik ha wol goed sjoen hear, mar nee, dat ha ik net sjoen yn elk gefal.
En as jo, ja, mar as jo nachts en jo sliepe, ha jo dan ek bot jokte en dan met name om je anus hinne?
Nee, no, wolris wat, mar ik tink mear dat dat dan is, ja, net echt jokte, mear wat, ja, wol wat sear docht. Fan natuerlik fan ja, hieltyd nei de wc.
Ja, jo moatte natuerlik ek hiel faak nei de wc, hè.

Mar net dat jo tinke fan oh, ik jokje my dêr hast uh.
Nee, dat net hear, nee.
Dus ja, dan is der, dan is der foar my gjin oanlieding om te tinken dat it wjirmen wêze kinne.
Oké, nee, no goed. Dan ja.
Hè, dat kinne we natuerlik no noch noait helemaal útslute, mar op basis fan dizze klachten, soe ik echt tinke dat it echt komt, dat it echt in magedarmynfeksje is. Dus dat soe betsjutte dat de klachten ek fansels wer oergean moatte. Hè, want dat it ek echt net langer duorje mei as fjirtjin dagen, hè, binnen fjirtjin dagen moat echt jo.

Ja. Nee, presys. Mar ja, ik wie wol, ja, ik tink wol fan no, ik fyn fiif dagen al bêst wol lang. Mar jo sizze fan no, de klachten kinne ek noch wol twa wike, tot twa wike duorje.

It kin echt wol in goeie wike duorje en dan kin it ek noch wol in wike duorje foardat jo darmen wer helemaal folle binne en foardat alles wer is sa as it uh, dêrfoar ek wie.

It is foaral belangryk om te soargjen dat jo genôch focht binnenkrije.
Ja, ja, ik ha, no, wat nim ik no? Ik tink no, wat kofje ensa en ik tink no, in dikke liter wetter elke dei. Uh, mar ja, ik ha ek it idee dat it natuerlik der no helemaal trochhinne spielt. Dus ja, hoefolle moat ik dan drinke? Moat ik no ek ekstra wetter drinke? Of oare dingen?

Hè, troch faak nei de wc, en troch ek it oerjaan. Dus eigentlik moat der wol mear as in liter uh, hè, ik soe, myn advys soe seker wêze twa tot trije liter.
Och, jakkie.
En dan hoecht it net allinnich mar wetter te wêzen, hè, jo meie wol tee, kofje en ORS, hè, dat is ek hiel goed tsjin it útdrûgjen. Kenne jo dat?
Oh ja, dat is ek sa, ja. Ha ik wol fan heard. Dat nimme se wol as se op fakânsje gean ensa.
Ja, presys.

Dus dat is ek hiel goed. Wat bûljon, hè, mei in protte focht ferlieze je ek in protte sâlt, dus
Dat is wol in goeie.
Dus dat hâldt it ek wat minder goed fêst. Hè, dus wat bûljon. Mar soargje echt wol dat jo, no, twa tot trije liter binnen krije en dan it leafst wat yn lytse, no, lytse hoeveelheden. En bijvoorbeeld ek as jo krekt, as jo oerjûn hawwe, toch wer even in kopke wetter of even in kopke bûljon, sadat it focht ek fuortendaliks wer oanfolle wurdt.

Hè, en as jo gewoan fierder sûn ite en mei genôch fezels, dan uh. It mei altyd, as jo tinke fan no, dêr fiel ik my better by. Mar it helpt jo fierder net.
Oh, no dan hat it net safolle nut. Ja, nee, oké. Dan, ja. En is it toch, of no ja, ik ha wol alle fertrouwen yn jo natuerlik, mar ik tink fan ja, ik fiel it sa heftich, is it dan net goed om toch even nei it sikehûs trochferwezen te wurden? Omdat se dêr toch even fierder noch ûndersykje wat it is, foar de sekerheid?
No, ik soe it, ik soe it eventsjes noch in pear dagen ôfwachtsje. Hè, it moat echt wol opknappe oer in pear dagen, en as jo tinke fan no, ik fertrou it dan noch steeds net, dan meitsje we gewoan even opnij in ôfspraak en dan kinne we altyd even fierder sjen. Mar op dit stuit sille se ek yn it sikehûs net mear dwaan.
Nee. Nee, oké. En uh, foar thús, wy ha wol twa wc's ensa. Mar moatte we noch, moat ik der noch om tinke dat, dat ik myn partner net besmet ofsa? Of kin dy dat net oernimme?
No, it is echt in baktearje, dus yn dy sin.
Gjin firus natuerlik, mar.
It is natuerlik altyd, nim altyd goed de hygiëne yn acht natuerlik, hè, mar jo hoege der net fierder bysûndere maatregelen, jo hoege net elk in eigen wc.
Oké. Oké, nee, dus dat is net, net sa as mei covid sis mar.

Oké. Nee, dan, no, dat is moai. Ja, no ja, dus net uh, it is net fijn, mar ja, dan moatte we mar tinke dat it toch wol oergean sil.
Ja. Ja. No, en jo meie altyd wer belje, hè, as jo oer in pear dagen tinke fan no, ik fiel my toch, of it slagget echt net om it focht binnen te hâlden.

Hè, we moatte natuerlik wol foarkomme dat jo útdrûgje.
Bin ik toch wol bang foar hear, dat ik wat útdrûgje. Ja.
Hè, dan meie jo altyd wer even belje, meitsje we wer even in nije ôfspraak. En dan sjogge we dêr even nei.

En de folgjende kear toch mar nei in oar restaurant.